Goeiemiddei.
Goeiemiddei. Ja, no ja, no bin ik hjir, want ja, uh, in wike lyn, toen ha ik in ûngemak hân.

Ik bin skilder. En no ja, ik stie op 'e trep, en ja, je witte wol dat je eigentlik net te fier oerrikke moatte, mar op in gegeven momint ja, ûnder it fervjen, en mar oerrikke en mar oerrikke en op in gegeven momint, ja hear, dêr klap ik del, mei de ljedder.

Dat soe bêst kinne. En dit is dus in wike lyn gebeurd.

En fan hoe heech ôf binne je fallen?
No, in meter as trije wol. Ja.
In meter as trije, dat ha jo noch knap dien. En je binne net bûten bewustzijn west?

Dat kin ik begripe. En je ha helemaal gjin wond?
Uh, nee, it kaam as it ware.
Want hiene je in pet op ofsa?
Ik hie gjin pet op, mar it wie blykber sa geunstich dat der gjin wond ûntstien is, mar omdat it is op it hier, op it stik fan 'e holle mei it hier derop, wie it. Ja.

No ja, wurch en no ja, iedere kear dy pineholle, dus ja, dan sliepe je ek freeslike min. Hè, want dy pineholle, ja, dan wol it net yn sliep falle.

No ja, je nimme dan iedere kear mar wer wat, hè, tabletsjes, aspirine. Uh, no ja. Dat helpt wol wat, mar ja, je bliuwe mar oan dy aspirines fansels.
Ja. Uh, en je klinke op dit momint goed, helder en allert. Kloppet dat?
Ja, dat is wol sa. Mar ja, it is wolris sa dat ik my ek wol wer ris wat draaierich fiel. En dan tink ik fan no, it is hast op it mislike ôf en ja, ik ha, no twa dagen lyn, ha ik ek ja, boppe de wc hongen te koarjen, hear.

Nee, omdat ik sa mislik wie. Sa, ja mislik en draaierich, ja wie ik toen. Ja.

Oké. Dat is belangryk foar my om te witten namelijk. En as je fierder dy pineholle in sifer jaan moatte fan ien tot tsien, ien is niks en tsien is ongelooflik hevige pine.
No, dan sit it wol op sân, acht.
Oké, dat is best wol in reedlik heech sifer.

En is dat mei of sûnder pynstilling?
Dat is as ik dan noch niks nommen ha, mar sjoch, as it dan sa mâl wer is, dan pak ik gau wer aspirine, want ja, dat wolle je leaver net de hiele tiid fiele fansels.
Nee. En dan sakket it wol ôf?
Dan sakket it wol ôf, ja.

Ja, no ja, uh, ja, dat is eigentlik ien kear gebeurd, ja.
Oké, dat falt ta gelokkich. Uh, en is der ek sprake fan geheugenferlies, dat je tinke fan, ik bin hjir en dêr in stikje fan myn film kwyt?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

Nee, en it is wol sa dat ik, no ja, as it hiel ljocht is hè, of fûl ljocht of in soad gelûd, in soad herrie, ja, dêr kin ik no min oer. Dus dat probearje ik safolle mooglik te mijen.
As ik it sa hear, klinkt it in bytsje of ha je in harsenskodding. Mar ik bin natuerlik gjin arts, mar no sjoch ik yn jo dossier, jo ha ek bloedverdunners?
Ja, dat kloppet, ja.
Uh, ja, de apaxiban kin ik stean sjen. Uh, liket my ek wol goed om even del te kommen dêrom. Want it kin natuerlik ek wêze, gean ik net fanút, hear, want jo rinne al in wike mei dizze klachten, mar soms kin der ek in bloedinkje ergens ûntstean en je binne fan trije meter hichte ôf fallen, dat falt ûnder in hoog energetisch trauma falt dat. Dat is wol reden om de húsarts even te besykjen en yn kombinaasje mei de klachten dy't jo ha, liket my dat wol goed om even it te litte tsjekken.
Ja, dat liket my seker ek oan te rieden, ja, ja.
En ja, foar de rest, mei in harsenskodding is it foaral belangryk, doch wol de daaglikse dingen foar safier't dat lukt. Uh, mar hâld wol yn 'e gaten, wat is mooglik.
Oké, dus je sizze net fan, uh.

Nee, mar je sizze dus net fan it is better om lizzen te gean of plat te gean.
Nee, dat hoecht net per se. Mar it is gewoan echt de basis fan de klachten dy't jo ha.

Uh, mar gean langsumoan wol troch mei de daaglikse dingen, mar fermij wol bijvoorbeeld it nei de telefyzje sjen, nei it telefoanskerm, dat is bêst wol hiel erch spannend, in protte prokkels krije je dêrfan binnen.
Ja, ja. Dat ha ik al fernaam, dêr ha ik freeslike hekel oan al, ja.
Ja. En ek mei fel ljocht fansels fan it skerm, liket my.

Ja, sil ik dwaan.
Uh, hoecht noch net op slach en stuit, want it akute is der wol ôf, want it is in wike lyn dus gebeurd.

Dus dat doar ik sa oan 'e telefoan no net, no ja, te sizzen, want it kin bêst wol even oanhâlde. Uh, mar ja, foaral, kom even del. Uh, ik ha om twa oere fan 'e middei, ha ik in plakje. Wat my betreft meie je dan wol even komme.
No, dan dogge we dat, ja.
Uh, stel, de situaasje feroaret no plots, jo krije echt in hiele hevige pineholle dy't je noch noait earder sa hân ha, uh, je reistje út 'e tiid, uh, der moat sowieso drekst belle wurde, desnoods fia de spoedlijn. En foar de rest, ha jo noch oare klachten? Ha jo noch lêst fan it of fan 'e bovenrêch?
Nee, nee, it is echt dy freeslike pineholle, uh, it is dat, no, sa no en dan dat draaierige en dat mislike. En no ja, sa't ik al sis, ek hartstikke wurch, want ja, je sliepe sa freeslike min, no.
Ja, kloppet. No ja, fan 'e middei, twa oere, sjocht de húsarts der eventsjes nei. En sa't ik sis, nimt it ta of begjinne je yniens hiel bot oer te jaan plots, dat is altyd in reden foar kontakt.

Nee, dat sil ik seker dwaan dan, ja.

No, foar no tankewol.
Sjogge we jo dan.